bûten adem wêze, jo ha krekt al ferteld dat jo yn it ferline covid hân ha.

Hoe sit it dêr no mei?
No uh, eigentlik, sûnt ik dy covid hân ha, ja, is myn enerzjynivo wol in hiele protte nei ûnderen gien. Uh, ja, in hiele protte saken binne net mear, kin ik net mear dwaan. Uh, ik wie altyd fanatyk oan it sporten en dat kin no net mear. Want ja, ik bin koartamich en ja, ik bin, ja.

En dat gie dêrfoar wol altyd goed?
Ja, nee, dat wie op sich gjin, gjin beheining foar my om alles te dwaan wat ik normaal dwaan wol, it wurkjen en dat soarte saken. Mar no, ja, somtiden, by de meast lytse saken stean ik al te hymjen. Uh, de treppen op en del en dat soart saken. Dat uh, ja, even nei bûten, no, dat giet dan wol, mar uh, ja. Net te fier mear, dus uh.
Ja, jo ha ek in fraach oft de klachten dy't jo no noch altyd ha troch covid binne.

Dat is wol, dat binne wol kenmerken fan longcovid. Dus it is, der sit, it is net de astma wêr't jo no lêst fan ha. En ja, it is wol sa, minsken mei astma binne der wol gefoeliger foar dan minsken sûnder astma. It is net dat it folslein los derfan stiet. Mar it is yn jo gefal is it wol folslein oan de longcovid, dat jo dêr lêst fan ha.

It liket in bytsje dûbeldop op dit stuit, hè, it hat beide mei de longen te krijen. Dat uh, is ja.
No ja, de astma is faak mear uh, in reaksje op yts en longcovid is ja, binne, dat is de skea dy't troch covid oanrjochten is, dy't net mear better wurdt.

En we sizze, it is wol hiel pittich, do komst der net mear echt fanôf.

It sil wol, it sil de hiele tiid by dy bliuwe.

Ja. Om te sjen, ja, ik hear it ek wol om my hinne natuerlik. Der binne folle mear minsken dy't ek longcovid ha, en dy ha eigentlik deselde problemen as wat ik ha. Uh, ik wit ek dat der in hiele protte ûndersyk dien wurdt uh, ja, it is eigentlik in nije soart sykte, dus it soe moai wêze as ik dit, ja.
Uh, in bloedûndersyk, dat uh, is net echt needsaaklik eigentlik om dat te dwaan by longcovid, omdat dat in besteand yts is. Mar om oare saken út te sluten, sa as in gronyske longûntstekking of uh, ja, wat siet dêr ek alwer, tyfus út te sluten, kinne we wol, is it wol mooglik om in bloedûndersyk te dwaan. Dat sil ik dan oanfreegje en dan sille we sjen nei ûntstekkingsmarkers en dan krije jo berjocht fan Certe, wêr't jo komme moatte, dat hjir yn Ljouwert sit, dat by de grutte glêzen piramide foarnaamlik. Dan sille jo dêr delkomme moatte en dan wurdt der gewoan in lytse nulle yn de binnenkant fan de earm stutsen en dan wurdt der in lyts buiske bloed ôfnaam.

Nee, nee. Moai.
En uh, ja, jo woene ek graach in foto fan de longen ha.
No ja, dat liket my wol uh, ja.
Ja, dat is ek, dêrmei kinne we ek, mar ja, omdat jo op dit stuit net lêst ha fan koarts of oare klachten, allinnich waarm wêze, kinne wy wol in longfoto meitsje, mar dy sil, dêr sil wol ienige wachttiid foar sitte omdat it net echt urgent is.

As jo bijvoorbeeld net te grutte ha. En jo hiene ek noch fragen, wat jo deroan dwaan kinne om de klachten te ferminderjen. Dat is, ja, rêst nimme, net trochsette, mar gewoan wannear'tst, wannear't jo tinke, it wurdt wat dreger op it stuit, ik nim even pauze. Dan even bykomme en dan wer fierdergean.
Ja. Foaral net trochsette dus.
Net trochsette.

En ja, wat wol min is, it is wol yts dat foar de rest fan jo libben by jo bliuwt, it is net, ja, it is dreech om te sizzen, do komst der net mear, do komst der net mear gau boppe-op.
Foar de ynformaasje dy't we op dit stuit hawwe.

Liket it dêr op, inderdaad.
Liket it dêr gewoan op.
Salang't dêr net goede medisinen foar binne.
Mar it is wol sa, faaks, faaks yn 'e takomst, kin it wêze dat der miskien wol wat fine dat jo wol helpe kin. Jo hiene al sein, binne der medisinen. Oft dy der binne. Dy binne der net spitigernôch.

It, ja, wat ik wol advisearje, is gewoan de medisinen dy't jo ha foar de astma te bliuwe brûken. Want wat it wol is, it kin elkoar wol fersterke, de, de longcovid kin de astma slimmer meitsje dan dat it is. Dus ik soe wol de pufkes bliuwe brûken.
Ja, nee, dat doch ik ek al hear. Dus uh. Ik fiel it ferskil wol tusken de astma en de longcovid, ja, dy binne gewoan ferskillend. It sykheljen dat uh, ja, dat hat dan te krijen mei ja, fermoeid bin.

Ha jo noch oare fragen?
No ja, ik wol graach wol meidwaan, meidwaan oan wittenskiplik ûndersyk ofsa. Witte jo oft der ek groepen binne, dy't? Wêr't ik my foar opjaan kin?
No, as jo dat wolle, dan kinne we der sawiesa wol even nei sjen oft de mooglikheden der binne. En as se der binne, ja, jo wiene hjirfoar wol altyd gewoan fit, want uh.

it sporten. Dus dat, dan binne jo wol inderdaad in goede kandidaat om, oft der ûndersiken binne, om dêroan mei te dwaan. Allinnich, it binne wol ûndersiken, we kinne neat belove.

Is it ek gefaarlik?
Nee.

De astma is uh, yn feite gefaarliker dan de longcovid sels.

En is dat ek te sjen op 'e, ast foto's makkest, datst longcovid hast? Of datst it hân hast?
Dat doar ik net te sizzen. Oft dat, oft dat echt te sjen is. Sjoch, we kinne faaks by uh, longontsteking of by COPD of by minsken dy't rikje, kinne wy it wol sjen, mar by longcovid kinne wy net sjen. Oft der daadwerkelijk wat is.

It sil, it sil earder de astma wêze dy't wy tink ik earder sjogge dan, dan de longcovid.
En is it ek sa dat de, dat ik op in gegeven momint ek wer siik wurde kin fan uh, fan de soarte fan covid noch dy't ik noch yn myn lichem ha? Of uh? Of krij ik it dan wer fan in oar? Krekt sayts as in gewoane gryp?
Fan wat jo no yn it lichem ha kinne jo sawiesa net mear siik wurde, want jo lichem hat antystoffen oanmakke tsjin de covid. En jo kinne wol fan oaren siik wurde, dan ha we it oer in krekt oare fariant fan covid dan dy't jo al hân ha, allinnich omdat it lichem wol it materiaal hat fan om te sjen fan hé, dit liket op covid, wurdst der wol minder siik fan dan oars. Noch oare fragen oer de longcovid?
Nee, ik tink dat it sa wol dúdlik is. Ja, it is spitich om te hearren dat it uh, dat ik der foar myn libben lang oan fêst sit, mar uh, ja, dat is dan net oars. En ik hoopje dat ik sels uh, dat ik wer normaal funksjonearje kin op in gegeven momint.
No ja, as jo dêr noch klachten fan krije, fan dat it oan de iene kant minder giet en it sit, dat jo net mear safolle, dat jo, ja, dat jo der in bytsje depressyf fan wurde, dan gewoan kontakt opnimme en dan kinne we sawiesa dêr wol wat foar regelje. En ik soe sizze, kalm oan dwaan, gewoan sjen, wêr binne myn limiten? Dêrnei ta wurkje en it kin wol wêze mei de hân de kondysje wat opbouwe, dat it noch wol wat better wurdt. Mar ik moat wol mei spyt sizze dat it net mear wurdt sa as fanâlds.
Nee, nee. Nee, no ja, dat sil ek wol wat problemen opleverje op it wurk. Ik bin no wol, se witte wol dat ik longcovid ha en uh, ik sit ek yn in spesjale wurkgroep om dy minsken, om mei inoar it ferhaal te fertellen sis mar en eigentlik ek in soarte fan dispensaasje foar it normale wurk bûten de regelingen dy't der binne. Dus uh, mar goed, uh, ja, dêr sitte se ek wol te sjen fan no ja, kin er wer oan it wurk? En wannear kin er wer oan it wurk? Uh, dus no ja.

Dat moat ik sels noch mar even útfine.
neame we dat. Gewoan goed útsykje wat wol en wat net kin.
Ja. Ja. Oké, no it is my dúdlik.

Tankewol.